Jo hienen ús belle, ik bin wykferpleechkundige, en ik begriep dat jo lêst ha fan de knibbel.
Ja, kloppet, ik ha behoarlik lêst fan de rjochterknibbel. It is stiif en sa no en dan ek aardich dik en read en dan kin ik him bijna net bûge.
Nee. Dat liket my hiel ferfelend.
Ja, dat is aardich lestich en pynlik.
En hawwe jo, at jo no sa troch de dei hinne sjogge, wat binne mominten dat jo it meast lêst hawwe?
It meast lêst ha ik at ik in poas stilsitten ha en at ik dan, ja, echt wol sitten. En dan wer oereinkomme.
Ja. Dus fanút rêst sis mar wer yn beweging komme, dat jout jo de measte pine.
Ja, dan is it stiif wurden en dan wol ik gean stean en dan is dat aardich pynlik.
En at jo dat no soenen moatte skoare, en wêrby't tsien echt ûndraachlike pine is en nul is gjin pine, hoe skoare je dan dy pine op dat momint?
No dan sit ik toch seker wol op seis, tink ik.
Oh ja. Ja, dat is bêst wol heech, hè? En at je no yn uh. Dus at jo wat faker yn beweging binne oer de dei, stel it is middeis, hoe sjocht it der dan út?
Ja, dan is it wol minder pynlik. Mar ik fiel it wol.

No, lit ik sizze, in trije, soms in fjouwer?
Ja, ja, presys. Kinne je ek voorbeelden jaan fan de daaglikse aktiviteiten dy't jo hawwe wêrfan't jo tinke no dêryn belemmert my de pine wol echt? Dêryn belemmert it my om dy aktiviteiten út te fieren?
No, bedoele je echt it húshâlden? Of dingen rondom hûs? Of ek wol aktiviteiten yn de frije tiid?
No, eiglik alles.
Uh, no myn man en ik hâlde der erch fan om sneintemiddei te gean rinnen yn it bosk.

En dat dat, ja, en dan it liefst in flink ein.

En dat is lestich mei in pynlike knibbel. En, ja, sa yn hûs, ja de treppen op, is lestich, ja alles wêr't ik de knibbel by moat bûge.
Ja presys. Ja. Binne der dingen dy't je helemaal net mear kinne dwaan?
No, ik bin wol in aardige taaie, dus ik set wol troch, dus der is op dit momint noch niks dat ik net kin. Mar as it erger wurdt, dan, dan komt der wol in momint dat ik bepaalde dingen net mear kin.
Ja. En hoelang hawwe jo dizze klachten al?
Uh, ik tink ûngefear in healjier.

Uh, ja, at it read en pynlik is dan lis ik der wolris in coldpack op.
Ja. As in kâld doekje sis mar, sa oer de knibbel?
Ja, dat is sa'n ding datst yn de friezer kinst stopje. En dan moat der inderdaad in doekje op de knibbel sadat it iis net fêstplakt oan de knibbel. En dat komt it, dêrmei nimt de swolling ek ôf. En dat helpt op dat momint, ja, wol wat.
Ja, presys.
En at ik erch lêst ha, of ik wit dat we in ein te rinnen gean en ik wol foarkomme dat ik erge pine krij, dan nim ik wol paracetamol.
Oh ja. Ja. Brûke jo elke dei paracetamol?

Uh, ja mar dat is al hiel lang lyn. Ik ha froeger frij aktyf follyballe. En toen ha ik ek wol meardere kearen lêst fan 'e knibbel hân.
Ja, presys. Ja. Binne jo al by de húsarts west mei dizze klachten?
Nee, noch net.
Nee, presys. Wêr tinke jo sels oan? Wat it soe kinne wêze?
Ja, ik wit it net sa goed. Want dizze pine is echt wol oars dan de pine dy't ik dan froeger wol oan koe ha. Ja, it is gewoan stram en stiif, dus ik tink wol dat it yts mei it âlder wurden te meitsjen hat.
Ja, ja, ja. It soe ek bêst kinne wêze dat it slitaazje is yn de knibbel. It sliten fan it kraakbeen yn 'e knibbel, sis mar. En dêrtroch kin dy pine ek ûntstean en dat hat inderdaad wol te meitsjen mei de leeftiid. En wêr't it ek mei te meitsjen kin hawwe is oerbelêsting, dus at jo swier wurk dogge of hawwe dien, of dat jo eardere blessueres hawwe hân en it kin soms ek wol wat erflike aanleg wêze. Herkenne jo dat? Herkenne jo dêr yts yn?
Ja, erflike aanleg, ik geloof net dat der yn ús famylje dit soart klachten foarkomme, tenminsten in kin my net herinnerje dat myn âlders dit, hjir lêst fan hienen. Ik doch gjin swier wurk, ek noait dien. No, tuerlik ha ik wolris in wat swierder kluske dien, mar ik ha in kantoarbaan wêrby't myn knibbel net swier belêste wurdt. Dus ik soe it net, dus dêr soe ik de ferklearring net kinne fine.
Nee, presys, nee. At jo sjogge nei it sliepen nachts, hoe sjocht dat derút? Sliepe jo goed, wurde je wekker fan de knibbel?
No it kostet my wol muoite om yn sliep te kommen omdat ik wol toch wol aardich lêst fan dy knibbel ha. It fielt soms ek, ja, waarm en dik oan, wêrtroch't ik net yn sliep kin komme. En dan op in gegeven momint wol yn sliep fal. Ik wurd nachts ek geregeld wekker fan de pine.
Ja, ja. En wat dogge je dan?
Uh, ja ik probearje dan sa kalm mooglik te bliuwen. Ik ha paracetamol neist it bêd lizzen mei in gleske wetter en dat nim ik dan nachts yn de hoop dat de pine sa snel mooglik ôfnimt.
Ja, ja presys. Ja, wat je soenen kinne overwege is om, en yn it gefal fan de nacht want nachtrêst is natuerlik wol belangryk, om standert foar de nacht wol paracetamol te nimmen.
Foarôf al, bedoele jo.
Ja. Ja. Dat soene jo kinne probearje om te sjen oft jo de nachten wat better trochkomme, sûnder dat jo wekker wurde fan de pine.
No, dat is wol in goed advys, tink ik. Ik sil it ris in poas probearje.
Ja. Uh, ik hear jo fertellen oer wat jo graach dogge mei jo man, hè, dat rinnen yn it bosk, it rinnen is foar jo fijn. No lukt dat wat muoiliker, wat docht dat mei jo?
Ja, it fyn dat wol lestich want ik soe it toch wol graach dy wandelingen bliuwe meitsjen. En ik soe it wol lestich te verstouwen fine as dat straks net mear soe kinne.
Ja. Ja.
Dat fyn ik gjin prettig foarútsicht.

Uh, ik tink wol dat dat my verdrietig soe meitsje, ja. En ek wol gefrustreerd. Datst yts watst altyd kinnen hast, dat dat net mear kin.
Nee, nee presys. En hawwe jo minsken yn jo omgeving dy't yn sokke mominten steun kinne biede?
Ja, ik ha ek goed kontakt mei de buorren. We komme geregeld by elkoar oer de flier en dan prate we oer fan alles en dit is ek wol yts wêr't ik it mei de buorfrou oer soe kinne ha.
Ja, ja. Op it momint dat, brûke jo ek hulpmiddelen no? Op dit momint? By it rinnen?
Nee, op dit momint net. En hawwe jo in idee welke hulpmiddelen?
No, je soene kinne tinke oan it brûken fan in stôk of fan in rollator sadat je stabiler kinne rinne.

En ik tink dat ik dy rollator ek sa lang mooglik bûten de doar wol hâlde.
Ja, dat snap ik ek wol. Ja. Ja. Mar soms is it toch wol goed om te sjen fan, wat kin my op dit momint helpe, sadat ik net ek de oare knibbel oerbelêst. Want at jo de iene knibbel pine hawwe.
Ja, dat risiko is der natuerlik ek ja.
Dat kloppet. Ja. En, in earste advys soe wêze wat my betreft is om te sjen nei in ôfspraak mei de húsarts. Fan is it inderdaad slitaazje fan it knibbel of is it wat oars. En op it momint dat it slitaazje is dan soe de húsarts jo troch kinne ferwize nei in orthopeed.

Ja, se meitsje inderdaad foto's, mar se sjogge ek hoe beweechlik is de knibbel en hoe, watfoar klachten hawwe jo presys en wannear, dus eiglik dat soart fragen dy't ik ek steld hawwe, dy sille jo dan ek wer kinne beäntwurdzje en dan meitsje se in kompleet byld fan wat is der presys oan de hân mei jo knibbel. Jo bedoele dan wol by de orthopeed hè?
Ja, ik gean der fanút dat de orthopeed de röntgenfoto makket.
Ja. En at dy fêststeld hat dat it slitaazje is dan komt dy ek mei in advys fan wat mooglike opsjes binne foar jo om de pine te ferlichtsjen en dat soe ek kinne wêze dat it in nije knibbel wurdt. Dat betekent dus in operaasje. En at dat it perspektyf is, dan wurde jo útnoadigd foar in foarljochtingsbyienkomst yn it sikehûs. Dan komme jo vervolgens op de wachtlist en dan wurde je ynpland foar in operaasje.
En hoe swier moat de slitaazje wêze om yn oanmerking te kommen foar in keunstknibbel?
No, dat wit ik net presys mar dêr kin de húsarts jo wol mear oer fertelle. Mar op it momint dat de pine jo sa belemmert yn it daagliks, yn it dwaan fan de daaglikse aktiviteiten, dan is dat wol in serieuze overweging oft jo yn oanmerking kinne komme foar in keunstknibbel.

En in operaasje is natuerlik net samar wat, der sitte ek wol wat komplikaasjes oan fêst, it. It kin wêze dat der in ynfeksje optreedt, fan de wond fan de operaasje. It kin ek wêze dat it lichem it net helemaal akseptearret, dus dat dy los kin litte. En dat binne ek goede dingen om dat te besprekken mei de arts. Mar it voordeel fan in keunstknibbel, at it echt wol sa fersliten is, is natuerlik dat jo wer mobiler binne en dat jo minder pine, gjin pine, minder pine hawwe. En sa'n keunstknibbel giet ek wol even mei, dat kin wol fyftjin of tweintich jier meigean. No, dan binne jo al in hiel ein.
Ja, dan bin ik al in ein op wei. Ja.
Okee. Binne der noch dingen dy't we noch net besprutsen hawwe, dy't jo wol graach soene wolle besprekke?
Uh, nee. Ik soe it sa gau net witte. Ik freegje my ek ôf oft der noch termen binne dy't we noch moatte beneame. Dy rondom dit tema belangryk binne.
Ja, stiifheid hawwe we wol sein, startpine hawwe we it wol oer hân. We hawwe it oer de nacht hân. Jo wolle graach wer goed kinne rinne, miskien ek wol fytse of licht sporte. It is ek wol belangryk om de oare heup of knibbel gesond te hâlden, troch beweging en de juste hâlding en miskien ek wol te sjen nei jo gewicht. Dan ha ik der noch wat yngoaid, hè?